Goeiemoarn, dokter De Jong.
Goeiemoarn, hear De Boer. Jo kamen fan 'e moarn by my op sprekoere, want jo ha wat klachten hearde ik fan 'e assistinte.
Ja, kloppet, ja.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 Uh, dus dat woe ik wol even mjitte litte. Uh, mar ja, ik ha ek, ja, in soad lêst fan hertkloppingen foar myn gefoel. Uh, ik fiel it hert faak wat bûnzjen en dan ha ik ek, ja, wol pine op it boarst. Dat jout my toch wol in lyts bytsje, ja, wat in eangstich gefoel. Uh, der sitte ek wol wat hertproblemen by ús yn 'e famylje, oan ús memmekant. En ik ha tsien jier lyn, ik bin no twaënsechstich, mar tsien jier lyn ha ik in hertynfarkt hân. Dat giet je net yn 'e kâlde klean sitten sis mar. Ja, ik fiel my faak wat koartamich, ik ha wat lêst fan koartamigens. Uh, no wolris wat draaierich en ik bin dizze wike twa kear flaufallen. Ik swit in soad, ja, ik bin wurch. Ik tocht, dit, dit kin net mear, dus ik, ik moat mar even del en sjen oft der wat serieus oan 'e hân is of dat ik my oanstel.
No, foardat we dan even fierder prate, dan gean ik earst even jo bloeddruk opmjitten. Uh, dan witte we alfêst wat dat is. Uh, en ik gean jo hertslach even mjitten, uh, dat doch ik drekt even, want hoe langer wy prate, hoe heger oft dy wierskynlik wurdt.

Uh, dus dan doch ik dat earst even. Ja, jo ha inderdaad wol wat in hege bloeddruk. Uh, hy is hûndertsantich om hûndert. Uh, dat kin ek bêst wol wêze dat jo dêrtroch uh, ja, wat eangstich binne. Uh, jo hertslach is op sich wol hiel erch rêstich. Dus dat is in goed teken. In bloeddruk is natuerlik noait bedoeld dat it altyd mar itselde is. Uh, jo sizze fan ja, ik fiel my net lekker, ik ha wat druk op it boarst. jo hawwe skiednis fan in hertynfarkt, dat allinnich al kin derfoar soargje dat jo bloeddruk omheech giet. Uh, jo seinen dat jo flaufallen wienen. Of hoe. Of hoe gebeurde dat?
No, de earste kear wie, wie ôfrûne moandei. Ik kaam út wurk, ik bin learaar, uh, ik wurkje op 'e middelbere skoalle hjir yn ljouwert. En ik fyts nei hûs ta, it wie wat, no, in lange, lange dei west, ik moast lesjaan oant healwei seizen. Ik hie foar it lêst, no, wat iten om, om tolve oere. Ja, doe kaam ik thús, in healoerke fytsen, en ik stapte fan 'e fyts, no, foardat ik it wist lei ik plat op 'e grûn en stie myn soan by my en dy besocht my wer wekker te meitsjen. Ja, en justermoarn barde it foar de, foar de twadde kear en doe, doe wie ik gewoan thús en der wie net echt wat spesjaals oan 'e hân ofsa. Doe tocht ik wol, no, dit is wol reden om in, om in ôfspraak te meitsjen.
Ja, no dat is it seker. Uh, justermoarn barde it ek. Uh, kamen jo doe krekt fan bêd ôf of pakten jo wat fan 'e grûn ôf, of?
Nee, ik die niks bysûnders, ja, ik hie in stikje bôle iten, myn brochje, no, foar de telefyzje op 'e bank en ik stie op en ik foel, ik foel wer del.
Oh, dat is net, en waarden jo ek uh, swart foar de eagen?

Of begûnen jo earen te sûzjen?

Beide. Uh, meastentiids binne dat soart klachten, ha net sa sear te meitsjen mei in hege bloeddruk, mar júst dat er wat te leech is.

Uh, op it momint dat jo draaie of stean gean, ja, der moat yn dy boppekeamer bloed wêze, mar ek yn jo grutte tean, en it hert kin dat eventsjes sa gau net oan. Uh, it is wol hiel belangryk om dêr rekkening mei te hâlden. Uh, ha jo thús ek in bloeddrukmjitter?

Nee, oké. No, jo kinne wol eventsjes ien fan ús meikrije. Uh, om te sjen fan ja, wat docht dy bloeddruk no, hè, oer de dei hinne.
En hoe doch ik dat, hoe mjit ik dat?
Uh, jo meie dat twa kear deis mjitte. Uh, moarns uh, in kear en it leafst net as jo krekt fan bêd ôfkomme en nei beneden strûze en de klean oan dogge en jo bôle pakke, uh, mar as jo even rêstich sitte te iten. En dan mjitte jo dy bloeddruk even trije kear achter elkoar mei trije minuten dertusken. Uh, dat apparaat dat wy hawwe, dy docht dat automatysk en dy makket dêr ek in gemiddelde fan. Uh, en dat dogge jo, hè, tolve oeren letter, dogge jo dat noch in kear op dy manier. Ek trije dagen achter elkoar en dan meie jo de assistinte dat wol even maile. Uh, dat seit my namelijk mear dan sa'n bloeddruk op dit stuit. Uh, ik ha yn jo medisynlist sjoen, jo krije ek al medisinen foar de bloeddruk en bêst wol folle. Uh, wannear binne jo foar it lêst te bloedprikken west?
Ja, ik tink twa jier lyn.
Twa jier lyn. Want jo binne noch wol by in kardiolooch ûnder behanneling?
Uh, nee.
Dat net mear, oké. Dat is ôfsletten destiids?
Ja, ik ha doe, ik tink fiif jier ofsa, noch ûnder kontrôle west en dêrnei, ja, ien kear yn it jier kom ik noch foar kontrôle, mar oars, oars net mear. Net standert alle moannen ofsa.
Nee, oké. No ja, it is op sich wol hiel normaal dat in kardiolooch dat, hè, ôfbout en op in gegeven momint ek seit fan ja, it is goed genôch. Uh, de lêste kear by de kardiolooch wie er tefreden lês ik yn 'e brief fan 'e spesjalist, dus dat is hartstikke moai. Uh, ik sjoch wol dat de medisinen dy't jo krije, dat dy der wol foar soargje, dat dy echt wol dy dips jaan kinne.

Uh, en it is even de fraach fan uh, ja, dogge dy, komme dy dips fan dy kombinaasje oan medisinen, dat it dêrtroch gebeurt, of is der yts mei de faten oan 'e hân. Uh, dus dat jo sels even bloed, uh, bloeddruk mjitten gean en ik ferwiis jo even nei it sikehûs om bloed te prikken. Uh, dat kin ús eventueel al wat mear ynformaasje jaan oer wat der no geande is.
Ja, oké. Jo sizze, it flaufallen hat wierskynlik neat te krijen mei de lege bloeddruk, mar jo metten krekt myn bloeddruk, doe wie er toch wol heech. Wat is normaal eins? Wêr moat ik, wêr moat ik oan tinke dan?
No, jo ha earder in ynfarkt hân, uh, en ek de kombinaasje oan medisinen, soe dy bloeddruk sa tusken de hûnderttritich, hûndertfjirtich, mei in ûnderdruk tusken de tachtich en njoggentich wêze moatte.

Dat soe it bêste wêze.

Uh, wat ik krekt al sei. Ja, jo binne, jo binne wat eangstich, eangstich om wat west hat en wat miskien komt, uh, en dat makket wol dat dy bloeddruk hiel erch eksplosyf wêze kin. Hè, stress soarget dêr echt wol foar. Dus it is, ja, hy is no heech, mar it is net te sizzen dat dat altyd sa is.
Nee. Nee, en dat gefoel fan dat bûnzjen, uh, en dy pine op it boarst dy't ik ha, en dy koartamigens. Wêr tsjut dat op, tinke jo?
It is, wannear ha jo dat gefoel fan koartamigens en dy druk op it boarst? Is dat as jo samar sa foar de telefyzje sitte, of is it foaral as jo wat dogge?
Ja, it is ûnregelmjittich, it kin beide. It is, uh, ik ha it wol, ik ha it wol as ik gewoan thús inderdaad telefyzje oan it sjen bin of as ik op bêd lis ek wol, mar net standert. En ik ha it ek as ik nei wurk ta fyts of as ik foar de klasse stean, mar ik ha der noch net in patroan yn ûntdekke kinnen.
Nee, oké. Uh, dan is it tink ik wol ferstannich dat jo in holterûndersyk krije. Uh, dat betsjut, jo krije plakkers op it boarst en der komt in kastje oan jo rym. En dat kastje registrearret fjouwerentweintich oeren achter elkoar jo hert. Uh, boppedat, as jo fiele dat dat hert op hol slacht sis mar, dan kinne jo op in knopke drukke. Dan registrearret dy dat ekstra. uh. Oan 'e hân dêrfan, hè, dat kastje, dat kinne jo wer ynleverje by de assistinte, dy koppelet him dan wer ôf. Wat hy registrearre hat, dat stjoere wy nei in kardiolooch, en dan kin dy dêr oan 'e hân fan dy, no ja, gegevens sjen fan hé, wat gebeurt der no? Uh, dus it is oan 'e iene kant dat kastje wat it registrearret, registrearret, en oan 'e oare kant, jo meie opskriuwe wat jo dy deis dien ha. Dus as jo inderdaad nei it wurk fytse, wol ik dat graach witte. As jo rêstich jo moarnsiten hawwe, wol ik dat graach witte. As jo foar de telefyzje sitte, wol ik dat graach witte. Want dan kinne wy sjen fan oké, wannear gebeurt it? En ja.
Dan kinne jo de aktiviteiten keppelje oan de mjitting sis mar.
Dat kloppet, ja, en seker ek as jo tuskentroch it gefoel hawwe dat dat hert sneller slacht dan as er slaan moat, uh, kinne jo op dat knopke drukke, en registrearret him ekstra.

Oké. No, dat is. En op watfoar termyn gebeurt soks?
Jo kinne daliks wol even by de assistinte lâns rinne om dêr in ôfspraak oer yn te plannen.

Nee hear, dat docht de assistinte, uh, jo meitsje in ôfspraak by har. Uh, jo krije in fiiftal plakkerkes mei triedsjes opplakt op jo boarst, sydkant en in diel fan 'e rêch. Uh, dat kastje wurdt oansluten oan 'e rym, dus it is wol handich dat jo even mei in rym om 'e broek hinne komme. Uh, en sa koppelet sy him ek wer ôf.
Oké, en hoe lang moat ik dat om hâlde?
Fjouwerentweintich oeren.

Kin ik dêr wol mei sliepe?

Oké. En moat ik, moat ik ek wer te bloedprikken, of sizze jo, jo binne twa jier lyn west en dat is genôch?
No, ik tink wol dat it even goed is om te dwaan. Uh, it is net sa sear dat ik ferwachtsje dat der hiele frjemde dingen yn sitte, uh, frjemde útslaggen, mar de kombinaasje fan medisinen, jo ha der ek in plastablet by sjoch ik. Uh, dy plastablet, dy hat, ja, it wurd seit it al, jo pisje mear. Mar wat dy docht, is it ôfdriuwen fan sâlt. Uh, hè, as jo tefolle sâlt yn je systeem ha, giet dy bloeddruk ek omheech. Mar troch dat medisyn kinne je júst ek tekoarten krije. Uh, en dy tekoarten, dêr kinne je je ek hiel erch naar troch fiele. Dus fandêr dat ik graach even wol datst te bloedprikken giest. Uh, en dan moatte we eventsjes sjen fan ja, is dat allegear binnen de wearden, of is dêr ek noch in reden wêrom oftsto dy net lekker fielst.
Oké. Ja, dat liket my goed dan. Uh, ja, ik siet ek al in pear kear te tinken fan ja, as it sa bliuwt, miskien moat ik dan wol in pacemaker, of is dat te fier yn 'e takomst, dat ik dêr no oan tink?
Ja, in pacemaker is, no, hast wol it lêste redmiddel. Wy ha gelokkich in hiel protte medisinen dy't derfoar soargje kinne dat dat hert langsumer tikket. En dêrneist binne der noch wol oare behannelingen mooglik, uh, om der ek foar te soargjen dat dat hert minder, ja, minder op hol slacht. Uh, om mei dy behannelingen te begjinnen, we kinne, as dat hert net wer it normale ritme oppakt, uh, en minsken sizze dan wolris tsjin my fan ja, dokter, it fielt wol of draaf ik de maraton, de hiele dei troch. Uh, dan kinne we jo ferwize nei it sikehûs en dan kinne se jo in klap jaan.

En dy klap, hè, dan krije jo, uh, pedals oan 'e foarkant en oan 'e achterkant, en dy klap dy soarget derfoar, of dy soe derfoar soargje moatte dat dat hert syn ritme wer oppakt.

Dat kin, of in kardiolooch, dy kin derfoar kieze om toch yn dat hert te gean en ierkes ticht te brânen, sadat dat net noch in kear gebeurt.

Dat binne wol, no ja, dan binne we al hiel wat stappen fierder.

Ik wol graach even sjen wat de útslach fan it holterûndersyk is. Uh, mocht dat sa wêze dat der toch regelmatich ûnregelmjittichheden yn sitte, dan soe ik jo in bêtablokker foarskriuwe kinne.
Wat is in bêtablokker?
In bêtablokker, ik lis it wolris út as, uh, de motor fan in auto, do joust gas, mar de bêtablokker is de poat op 'e rem. Hè, dus do kinst gas jaan watst wolst, mar dy poat, dy bliuwt op 'e rem. Dus hy, dat hert, dat kin net sneller klopje.

Uh, dat kin ek wol neidielich wêze, hè, want asto sporten giest of hiel fysyk beuzich bist, ja, hâldsto ek dy poat op 'e rem. Dat kin der wolris foar soargje dat minsken tinke fan oh bliksem, wat is dit? Uh, mar dêr moatte we dan even in modus yn fine fan ja, hoe fielt it en hoe giet dat dan?

Dit binne tabletsjes dy't frij snel wurkje. Uh, en dêr ha we bêst in hiel grut skala oan, dus faaks, yn 'e measte gefallen, ha minsken genôch oan sa'n medisyn.
Ja, oké. Uh, ja, ja, ik bin ek in stevige smoker, moat ik earlik sizze. En ik mei ek wol graach in slokje ha. No, ik nim ek wol in pear kear yn 'e wike, as ik earlik bin, in wyntsje, soms ris in buorreltsje. Uh, no ja, meastal trije, fjouwer glêzen op in jûn. Is dat in probleem?
No ja, jo ha krekt sels sein dat jo tsien jier lyn in ynfarkt hân hawwe en it liket my sterk dat de kardiolooch toen net sein hat dat it better wie dat jo ophâlde soenen mei roken.
Dat hat er wol sein, mar ik ha net harke.
Nee, jo ha net harke. Nee, dus dat is op sich wol in kar west dy't jo sels makke hawwe en wat drinken betreft ek, ja, we kinne natuerlik heus wolris in buorrel hawwe, dat hinderet niks. En ek wolris mear as ien. Mar as jo daagliks drinke en seker mear as trije glêzen, dat is wol in hiel grut probleem.
Ik drink net alle dagen, hear.
Net alle dagen.
Mar wol trije, fjouwer kear yn 'e wike.

Ja, dat begjint sneintejûn.
Dat begjint snein. Ik tocht earder tongersdeitejûns. uh, mar. Uh, mar dat is wol, seker de skiednis dy't jo hawwe, is dat natuerlik wol in hiel grut probleem. Uh, jo binne bekend mei hert- en faatsykten. En faatsykten en jo, ja, soargje der bêst wol foar dat de kâns grut is dat dat wer ris gebeurt. Troch it roken, troch it drinken fan alkohol. Uh, dus it liket my wol ferstannich dat dat, of wy der nochris in kear oer hawwe, of dat jo ris in kear nei de POH gean, de praktijkondersteuner, om it dêr ris in kear oer te hawwen fan wat, wat kinne we dêrmei dwaan?
Oké. Ja, dat is miskien wol, wol goed. Want no ja, ik wol net, ik wol net noch in kear in hertynfarkt ofsa ha, want ik fûn it strontferfelend. Uh, ik lis ek in hiel skoft út it wurk, en dat moatte we gewoan net ha.
Mar jo ha net echt dingen feroare. Dus it is wol hiel ferfelend sa lang as jo der gjin lêst fan hawwe.
Ja, sa lang't je der gjin, ja, mar sa lang't je der gjin lêst fan hawwe, dan is it fier fuort. No, dan fielt it net of dat it wer gebeuren giet, mar no't ik wat lêst krij fan klachten, tink ik oh blinder, ik moat toch wol wat feroarje bin ik bang. Ja, en wêr't ik ek wol in bytsje mei yn 'e holle siet, ik ha, ik ha fjouwer bern. Uh, kinne dy it ek krije, dy hertklachten? Is dat erflik, of, of hoege se hun noch gjin soargen te meitsjen?
Uh, no, we witte wol dat as, as, hè, jo wienen twaënfyftich, dus we witte wol, dat as jo foar jo sechstichste wat trochmeitsje, dat jo bern dêr wol earder lêst fan ha kinne, omdat it dan faak toch ergens genetysk wol wat sit. Uh, mar dat is it ek. Dat hat natuerlik ek te meitsjen fan ja, hoe't jo bern binne. Uh, hè, binne se sûn? Sporte se genôch? Binne se net oan it vapen? Hè.
Se libje wol sûn hear.
Se binne wol sûn.

Ja, no ja. Dat is natuerlik, dat is, dat is de grutste, no ja, dat is hiel erch belangryk. Hertkloppingen op sich binne net erflik. Nee, dêr hoege jo net bang foar te wêzen, nee.
No ja, myn soan, dy kaam lêsten al by my en dy sei, heit, krij ik dit ek? Mar dan kin ik him dus wol gerêststelle dat dat wol tafalt.
Jo kinne, ja, ja, jo bern binne in goeie tweintich, uh, dat binne net de leeftiden wêr't dit soart saken al begjinne te spyljen. Uh, de reden dat jo it trochmakke hawwe is, no ja, toch ek wol hoe't jo leefd hawwe, de ôfrûne sis mar fjirtich jier.
Ja. Ja, kloppet. Dan krije je no even de deksel op 'e noas, sa't se dat moai sizze.

Oké. No, dan moatte we no earst mar foar sa'n holterûndersyk en foar te bloedprikken en dan mar wer sjen tink ik, of net?
Ja, dat liket my in goed ding. Jo kinne daliks by de assistinte lâns rinne en dan dêr even in ôfspraak ynplanne. Uh, dan meie jo in wike letter de praktyk wol even belje foar dy útslach.
Oké, dat is goed.
Dat kinne jo sels wol even dwaan.
Oké, dan dogge we dat.
Dan hoech ik dêr namelijk net oer nei te tinken, dan leit dat by jo.
Ja, dat is goed. No, tankewol.
Graach dien. Ha jo oars noch fragen?

Ja, mocht der noch wat wêze, jo kinne ús altyd fia de mail ek berikke en dan krije jo dêr wol it antwurd op.
Is goed, dan dogge we it sa. Tankewol.
In noflike dei.